No, dokter, ik ha in bytsje, ik ha lêst fan myn linkerfoet eigentlik. It sit der wat ûnder. En ja, it wurdt hieltyd erger en no ja, it rinnen giet my net al te bêst ôf.
En hoe lang spilet dat no?
No, it is, ja, dizze wike begûn en nei in kuierjen of in stikje rinnen, dan pfoe, docht it my al sear. Ja, rjochts net, mar echt spesifyk hjir links.
Allinnich links?

Oké, en hoefolle meter is dat? Hast ienich idee?
No, dat is, no, wat sil it wêze? Trije-, fjouwerhûndert meter?

Ja, ja, dat, normaal wol, mar.

No giet it my net sa bêst ôf.
Nee. En do seist, it spilet in wike. Is der ek, is der wat gebeurd? Bist knoffele of uh, fallen?

In bytsje oerbelêsting ofsa, ik wit it net.
Hast ergens tsjinoan skopt?
Nee, net iens. En as ik gewoan rêstich sit, dan, no, dan bliuwt de pine ek wol hingjen eigentlik.
Oh, dat is wol hiel aaklich. Hé, en hoe is it ast moarns út bêd komst?
Ja, dan oan it begjin fan 'e dei is it noch reedlik, mar no ja, as ik dan beuzich gean, dan wurdt it, wurdt it hieltyd minder eigentlik.
Dus dan jûns, dan is it op syn slimst?

Hé, en uh, nimst ek pynstillers tsjin de pine?
Ja, ik, parasetamoltsjes nim ik wol, ja.
En helpt dat?
Nee.
Hielendal neat, of?

Nee. Ja, wol in kear in ferrekte ankel ofsa, mar dat is, dit fielt oars.
Dit fielt oars, dit sit mear oan 'e ûnderkant fan 'e foet.
Dit sit hjir echt by de hakke, ja.
Dus uh, oké. Goed, no, we moatte mar ris even, ik moat der mar ris even nei sjen. Meist beide sokken en skuon wol even útdwaan.

No, ik ha dyn fuotten krekt even besjoen, en it is mei name sis mar as ik oan it begjin fan 'e hak druk, dan docht it dy flink sear.

Uh, en wat we dêr sjogge, is sis mar, dêr start de peesplaat dy't fan 'e hakke nei de foarfoet rint. Uh, en dat is toch in soarte fan oerbelêsting, watst sels ek al seist, fan hé, ha ik net in?
Nee, it wie net in botsing ofsa, nee.
Overbelasting. Dus dat kloppet. Uh, hast nije skuon? Ja. Soms sjogge we mei nije skuon dat dy belesting oars is sis mar, en dat sa'n foet dêr echt oan, oan wenne moat. Uh, om dit patroan te trochbrekken, uh, moatst eigentlik soaltsjes ha allinnich ûnder de hakke. Want dan sjochst dat dy hakke uh, dy rint oars rjochttroch en ast in soaltsje ûnder de hakke dochst, dan is dy brekking fan dy peesplaat krekt in bytsje oars, is dy belêsting oars, en dan herstelt it. Uh, dy soaltsjes, dy moatte wol ûnder beide hakken, want oars giest bryk rinnen en dan komst hjir oare wike mei ik ha it yn 'e rêch.
Ja, dat moat ek mar net.
Dus it moat wol ûnder beide hakken, want oars dan krije we oare problemen. Dy gelsoaltsjes, dy moatst sels keapje. Dy ha se te keap by de Kruidvat, by de Scapino, ek by de hiele djoere skuonwinkels. Dêr kostje se kapitalen.
Oh ja, dat moat mar net.
Uh, ik ha it sels in skoftsje lyn hân, toen ha ik se by de Scapino kocht. Dêr kosten se in tientsje.
En dy dogge it ek?
Dy binne like goed as dy djoere soaltsjes dy'tst ergens oars keapest.

Dus ik soe seker, it binne gelsoaltsjes, dus lekker sacht, dus it feart ek in bytsje sis mar. Uh, de earste dagen wol it wolris wat slimmer wurde.
Oh ja, it moat ek wer even wenne seker.

Ja, ik kin wolris wat ûngeduldich wêze, ja, ja.
Juist, dus dan, dus sis mar, in dei of trije sjochst soms, net altyd hear, mar dat it in bytsje slimmer wurdt. By de measte minsken bliuwt it min of mear gelyk en dan sjochst nei, no, nei ien, twa wiken, begjint it op te knappen en dan nei trije, fjouwer wiken, is it faak wer klear.
Even geduld ha.

Dus in wike sis mar moatst it echt even besjen en dêrnei ferwachtsje ik in steigende lijn.
En dy soaltsjes kinne myn gewicht ek wol hâlde? Ja, ik bin wat oan 'e swiere kant, mar.
Dy soaltsjes, dy kinne dyn gewicht prima hâlde en uh, sjoch, foar ús fuotten, dy moatte ús gewicht meidrage. Dus uh, as we wat minder swier binne, ha ús fuotten it ek minder swier, dan ha se it lichter. Mar dit hat neat mei dyn gewicht te krijen. Dit is gewoan pech. Dus uh, no is it wol sa, sis mar, dat minsken mei in wat oergewicht, dy ha op lettere leeftiid wol mear kâns om lêst fan 'e knibbels, fan 'e fuotten, fan 'e ankels te krijen, fan 'e heupen. Want ja, dat gewicht moat allegear wol meinommen wurde.
Ja, presys, dat hat myn heit no ek, dat gedonder. Ja.
Ja, hat er slitaazje yn 'e knibbels?
Ja, dy is ek net sa licht. Ja, it is wat erflik hè, mar ja. Dy hat der ek wat lêst fan 'e knibbels ja.
Ja. Dus, en ast seist fan no, goh, dit is in oanlieding om toch ris deroer nei te tinken fan hé, soe ik net ris wat mei dat gewicht moatte? Ik tink dat dit in moai momint is, want dat gewicht, hoe langer oft we dat meislepe moatte, hoe ferfelender dat foar it lichem is fansels.
Ja, presys ja.
Want hast sels sayts fan ik soe der wol wat oan dwaan wolle?
Op sich wol, mar ja, hoe dan, hè?
Hoe dan. En hast der wolris wat oan dien?
No, ja, ik ha wolris wat besocht, om wat te sporten, mar dat wie goede foarnimmens, hè, oan it begjin fan it jier. En dan kinne je wol in abonnemintsje.
Yn febrewaris wie dat wer dien.
In abonnemintsje, mar no, ik hâld it net echt fol.

Dus ja, dat helpt ek net echt foar it gewicht.
Nee. De tredde helte, hiel belangryk, mar inderdaad, as je wat oan it gewicht dwaan wolle, dan binne de earste en twadde helte eigentlik belangriker sis mar. Uh, goed. Want hoe swier bist as ik freegje mei?
Uh, hûnderttweintich.
Oh, dat hie ik dy net jûn, mar dat is.
Nee, mar ik bin ek aardich lang, dus dat ferdielt it.

Ja, hoe lang bist?
Ik bin ien njoggentich.

Ja, wol ik wol leauwe, ja.
Dus, no sizze we altyd fan ast earst ris tsien prosint ôffalle kinst, dus as der earst ris tolve kilo ôf kin, dat soe al hiel moai wêze.
En moat ik dat allegear sels dwaan? Of kinne je wat help krije, of hoe?
No, dat is, hinget der in bytsje fan ôf sis mar, uh, oftst sels, ast oanjoust fan no, dit is it momint, ik wol der no wat oan dwaan, dan kin ik in ferwizing foar dy meitsje en dan dogge we dat nei in GLI-programma. Dat is de gecombineerde leefstijl interventie.
Ja, ja. Djoere wurden, hear.
Ja, dat binne hiele djoere wurden. Ja. Witst, dy betink ik ek net. Uh, en ik ha der ek net in oare term foar, sa hjit it sis mar. It wurdt fergoede troch de soarchfersekerder en uh, watst dan dochst, dan giest, is it in kombinaasje. Gecombineerd, seit it al, hè. Dan. Giest nei in diëtiste ta, dy giet mei dy sjen fan hé, hoe sit it mei dyn iten en drinken en wêr is noch winst te beheljen? of wat kinst oanpasse dêryn? Mar it is ek in sportprogramma, dus it is en wat dwaan oan it iten en drinken, en wat dwaan oan bewegen. Uh, de teory fan ôffalle is namelijk hiel maklik. Je moatte mear kaloryen ferbrâne dan dat der ynkomme. Dat, op papier stelt it neat foar. Mar yn 'e praktyk wurket dat oars. Uh, dus ja, mei dat bewegingsprogramma giest natuerlik mear ferbrânen.

En mei de diëtist giest sjen fan hé, hoe kinne we wat oan de intake dwaan? No ja, en as der natuerlik de intake wat omleech giet, it ferbrânen omheech, ja, dan giet it gewicht nei beneden.
Ja, dat is in hiele keunst, ja. It wie altyd sa fan as ik dan ekstra yn beweging kom, dan krij ik ekstra honger, en dan giet in skaaltsje brún fruit giet der wol yn.

Mar ja, no moat it even.

Ik wurd ek âlder, dus dat skeelt ek, ja.
Dan moatte we miskien in oare foarm fan fruit útsykje.
Ja, presys ja.
Dus uh, mar dêr sil de diëtiste mei dy nei sjen fan hé, ast op sa'n momint honger krijst, wat binne goeie produkten om wol te nimmen?
Ja, presys. Dêr witte se fan alles fan, ja.
Ja, want it is fansels net de bedoeling datst honger lijst. Dat hoecht echt net. Dy tiid, dat we minsken op sa'n strang dieet setten dat se de hiele dei honger hienen, dy ha we echt hân. Dus bewege is echt folle belangriker. Uh, en dêrom dogge we de kombinaasje dêrfan. Uh, en dêr ha we echt hiel goede, goede resultaten mei. En.
No, moai dat se dan helpe kinne dêrmei, hè?
It is wol sa, it giet net hurd. It mei in crashdieet, dus dat is gewoan net ite, dan falst hiel rap ôf, mar dan sjochst ek, it sit der noch folle sneller wer by en faak ek in pear kilo ekstra. En dan komst yn it jojo-effekt. Mei dit programma giest stadichoan, giet it gewicht nei beneden. It gewicht giet net allinnich nei beneden want witst, no is it foaral ek in protte spek, straks krijst mear spieren troch dat bewegen. En spieren binne wat swierder dan fet. Dus dat gewicht sil net gau nei beneden gean, mar dyn lichem wurdt wol folle sûner, omdat dat fet fuort is sis mar. Uh, en no, witst, ik bin sels fyftjin kilo lichter wurden. En it skeelt sa'n ein, dêrnei. Dêrnei wurdt it bewegen ek leuker, want it wurdt namelijk steeds makliker.

Dus uh, en as it makliker is, dan dochst it ek, ek sneller. Want no is it gewoan ek te swier om it te dwaan, dus dan tinkst al fan, foardatst deroan begjinst. As der wat gewicht ôf is, wurdt it hieltyd leuker.
No, as ik dan wer ris wat ha, dan giet it herstel dus ek wat better.
Oer it algemien wol, ja.

Nee. It is sis mar, it herstel sil net sneller gean mei dit gewicht. Mar it wurdt der net erger fan.

Ja, mei dy gelsoaltsjes.
Oh ja. Mar net, gjin medisinen of yts?

Dus dan moat ik gewoan even folhâlde.

Dus en ast nei fjouwer wiken tinkst, no, se kin it leuk ferkeapje, mar it jout my allegear neat, dan moatst wer komme. Uh, yn hiel slimme gefallen sette we der soms in spuit yn.
Oh ja. No, dan ha we dat noch achter de hân.
Mei in ontstekingsremmer, dus dat ha we achter de hân, mar dat komt echt net faak foar.
Earst mar even sjen hoe't dit giet.

No, dankjewol, sil ik dat even útprobearje.
Sukses, uh, en ik meitsje foar dy in ferwizing nei de GLI, dy sil ik dy maile en dan moatst sels dêr in ôfspraak meitsje.

En in hiel protte sukses dermei.
No, dankjewol.